Goeiemiddei.
Goeiemiddei. Ja. Ja, ik bin hjir omdat ik eigentlik, ja in hiel soad prûste moat. De hiele tiid. En, ja de eagen dy binne my sa read en it jokket sa, ik sit hieltyd ek mei de hannen yn de eagen, dat dogge je dan, dat witte je wol, dat moat net, mar dat dogge je dan al.

Nee, dat snap ik. En sinds wannear spilet dit sa?
Uh, ja eigentlik, no, yn lichte foarm wol in wike, mei dat prûsten en sa. En mei dy reade eagen en dat jokjen dat is no fan de lêste dagen.
Okee. Dus dat nimt wat ta. Binne je ek bekend mei yts fan heakoarts tafallich?
Nee, net dat ik wit, dêr ha ik eigentlik noait lêst fan hân. Nee.
No, as ik it sa hear klinkt it in bytsje as, yn ieder gefal, want it komt no bêst wol akút opsetten, je binne foar de rest net siik derûnder, gjin koarts?
Nee, dat is hielendal net sa. Mar, wol dat ik soms wolris, no ja, it wolris wat benaud ha, sil ik mar sizze. Dus dat it sykheljen wat muoilik is.

En dat je suver ek fine dat je, no ja, je fiele je wat benaud.
Ja. En dat is ek sinds dizze wike sa.

En is it dan hiel hevig, dat je tinke fan blikje, ik kin de trep net iens mear op rinne, of de wc is ek al swier om dêrta te kommen?
No, dat net sa sear. Nee, nee. It is wol dat je somtiden dan tinke, oh ja, it sykhellet swier, sa.

Uh, nee, want ja, it is eigentlik yts wat, ja, yn de famylje wol mear foarkomt. Dus dan is it krekt of is it gewoan. Mar ja, sa't it no is, fyn ik it te te slim, seker mei de jokte en mei dy reade eagen en sa, en, hè, dat bytsje benaude, en dat prûsten, dat ha ik al wol faker meimakke mar dizze oare klachten dy't der no by komme, dat is nij.
Ja, mar noch noait sels yts fernaam dus.

Nee. No, it klinkt as heakoarts, as ik it sa hear, en it komt dus ek wol yn de famylje foar sa't je sizze.
Ja, dat ha ik no wat op in oar momint, mar oars ha dy dêr ek it meast yn it foarjier lêst fan.
Ja. Koartste klap is eigentlik om dêr in antihistaminicapiltsje foar de nimmen. Histaminica dat is in stofke yn it lichem dat in allergyske reaksje dus jout en dit piltsje giet dat tsjin. Hoecht net op resept, kinne je gewoan sels keapje, by de Kruidvat bijvoorbeeld, loratadine. Uh, it gebrûk stiet op de ferpakking, hoe't it moat, en dat dempt faak de klachten. Stel, it helpt net goed, dan kinne je altyd even wer belje want der binne ek wol eachdrippen foar, der is ek wol noasspray foar, mar oer it algemeen is dit de earste stap om even út te testen fan hé, jout dit wat.
Okee. En helpt dit dan ek tsjin de jokte?

Dus echt it hiele lichem, net op in bepaald plak. Nee, it kin der tsjin helpe, soms kin it ek helpe om koalstof te smarren, dat ferlichtet it wat. Foaral soe ik sizze, de earste stap is in antihistaminicapiltsje.
Ik ha it yn 'e gaten. No ja, gelokkich is der wat foar.
Ja. Jout it dus niks, belje dan even want dan moatte we ek even fierder sjen fan, en no, hawwe we yts sterkers wat we ynsette kinne, of toch in noasspray, miskien ek in anti-allergieonderzoek fan hé, binne je allergysk foar pollen of foar oare dingen.
Ja, dat kin natuerlik. Ja.
Dus dat is tink ik foaral no belangryk en ja, miskien fierder onderzoek úteinlik, stel it is echt hiel hinderlik.
Ja. En, no ja, wat is de ynskatting, at ik dy histamine krij, hoelang oft it dan noch duorje sil?
Ja, sjoch salang't it heakoartsseizoen is, en de pollen dy binne der wêr't jo allergysk foar binne, ja sa lang sille jo der ek lêst fan hawwe. Dus ik hoopje gewoan dat it waar omslacht en it begjint te reinen. Dan hawwe je der minder lêst fan. Dan sweeft der natuerlik minder troch de loft hinne. Mar ja, in bytsje moai waar is ek net ferkeard.
Nee, dat is wol noflik. Dêr hat gjin ien beswier tsjin.

Mar wurde jo wol echt siik, belje dan wol gewoan. No ja, en hâld eventueel de ruten ticht, dan hawwe jo der yn 'e hûs minder lêst fan. Ik ha wolris earder minsken faseline ûnder de noas en om 'e eagen smarre, want dat hold dan de pollen tsjin, dat it net daadwerkelijk nei binnen ta giet.
Is ek in tip, is ek maklik te dwaan.
Sinnebril op, is ek noch in idee. En dus eventueel dy piltsjes even probearje om te sjen fan wat jout dat.
Ja, no dan sil ik dêr om fuort. En, ja, dan mar ris ôfwachtsje.
Ja. En gean no natuerlik sels noch net gersmeanen of yts dergelijks, want dan meitsje je it foar josels allinnich mar erger.
Okee. No, dat hoecht net sa faak, dus dat doch ik dan ek mar net.
Okee, dat is wol belangryk om te witten. Nee, dan, kinne jo dêr earst mei út de fuotten wei?
Uh, ik tink ik wol. Ja, ik helje dus dat middel, histamine, en dan sille we dat ris probearje en dan dy tip fan dy faseline dy sil ik ek ter herte nimme. Ja. Okee.